Goeiemiddei. No, ik ha lêst by it sykheljen, en it is in soad hoastjen en ja, dêr ha ik al in pear dagen lêst fan. En ja, stekken en oare dingen, it is ja, yn myn longen, mar ik bin toch ek bang dat it wolris ticht by myn hert kin komme. Dat it dêr miskien ek wol weikomt.
Dat klinkt ferfelend. Dat is it seker, ja.
Ja. En jo binne bang dat it miskien it hert is?

Ja, en hoe komt dat, dat je dêr benaud foar binne?
Ja, ús buorman, ja dy hat der ek altyd lêst fan. En dy, no dy kin helemaal niks mear. En no ja, en myn âlders, dy hiene ek altyd lêst fan it hert, en ja, nee, ik sjoch it oeral om my hinne, en dan silst sjen dat ik no ek oan 'e beurt bin.

Nee, dy binne beide al dea. Ja.

Oke, dus beide âlders oan it hert ferlern.

Oh, dy binne wol jong ferstoarn dan.

Dan snap ik jo soarch. Ja. En je ha it oer stekkende pine, sinds in pear dagen. Ha je ek wolris lêst dat jo druk op 'e boarst ha, krekt asof der in oaljefant op stiet?
Ja, dat ha ik hiel faak, ja.

En strielt it dan ek út nei de earm of de skouders of de kaken?
Ja, oeral, ja, oeral, ja. Oeral lêst fan.
Ja, oké, en ik wit net, sporte jo ek? Of? Hè, binne je aktyf beuzich?
Ja, in bytsje kuierje, dan doch ik toch noch in bytsje myn bêst. Mar ja, om no te sizzen dat it hiele einen binne, dat falt ek wol wer wat ta. Sa'n soad tiid ha ik der ek net foar.

Ja, seker, dan is it inderdaad of rinne der allegear oaljefanten oer my hinne. Ja, oer it hiele liif, ja.
Dat je noch leve.
Ja, dat freegje ik my ek wolris ôf, hoe't dat kin.
Ja, nee. En roke jo ek?
Ja, ek. Ja, ik rook ek noch.
Ja? Hoefolle per dei?

Ja, dat is ek al fyftjin jier, ja.
Ja, en drinke jo ek alkohol?
Ek, ja.
Ja? Hoefolle per dei?
Ja, in gleske of trije, fjouwer. Ja.
Ja, en is dat dan bier of wyn, of sterke drank?

Oké. En drugs? Brûke jo ek drugs?

En is dat dan wyt, of marihuana, of kokaïne, heroïne, xtc?
Ja, it is dan toch, no ja, as ik dan goed oan it roken en oan it drinken west bin, dan wurd ik altyd hartstikke wurch dus dan toch mar even in snúfke, no. Ja.
Ja, oké. Uh. En no't wy it oer dy drugs ha, brûke je ek wolris fia nullen? Of?

Oké. Dan wer werom nei dy druk op 'e boarst. Want ja, dat strielt dus oeral nei út en je binne wat benaud en je ha no ek dy stekken derby. Dus we moatte even sjen, ja, hat dat no mei mekoar te meitsjen of net? Hè, hinget dat samen? En as je hoastje, hoastje je dan ek slym op?

Ja? En watfoar kleur ha dy?
Dat is swart, ja.
Oké. Moatte je ek wolris spuie?
Ja, ek wolris, ja.
Ja? En is dat dan ek read of swart?
Alle kleuren, ja. Allegear stikjes, allegear ferskillende.

Ja, dy is goed. Ja.
Ja? En gean je elke dei nei de wc om te poepen, of is dat om 'e dei, of?
Ja, elke dei ûngefear, ja.
Ja. No, dan ha ik hjir in plaatsje, dat neame we de Bristol stool scale, dêr sjogge je eins foto's fan ûntlesting fan ien tot en mei sân. En ien, dat binne kninekeutels, sa't je sjen kinne, en sân is diarree, hiel tin. En dêr tuskenyn sitte allegear gradaasjes. Hoe sjocht jo ûntlesting derút?

Oké. En is it brún of giel of wyt of swart?
Ja, it is wat gielich, ja.
Oké. Wolris bloed of slym derby?
Ek, ja, ek, ja.
En is dat bloed dan read?
Ja, ja, dat is hartstikke read.
En ha je dat ek by ôffegen?

Ja, seker, dat moat ik ek, ja.
Oké. Ha je ek noch pinebúk derby?
Ja, ja, ferskriklik, ferskriklik, ja.
Ja. En merke je ek wolris dat je in kloppende swelling ha yn 'e búk?

Oké, no, dan gean ik even lichaamlik ûndersyk dwaan, meie. Je wol even alle klean útdwaan behalve it ûnderguod. en de sokken meie ek wol oan bliuwe. Uh, no, ik gean even fia in bepaalde folchoarder en no, jo prate gewoan tsjin my, dus de A is frij. Frij. mar as de a net frij is, dan kin it wêze dat ik of in pipende ynademing hear, hè, in stridor, of dat dy helemaal gjin adem mear hellet, of dat dy wat rochelet of reutelet. Mar jo prate tsjin my, dus dat is moai. No, by de B krije je in kniperke om 'e finger. Finger, dan sjoch ik even nei de saturaasje, it soerstofgehalte yn it bloed. No, dy is fiventachtich, dat is net al te.
Oei, dat is net sa moai.
Nee, en dan de hertslach is hûnderttweintich per minút. Mwoah. Dat fyn ik ek net hiel fijn. Dus ik fiel even oan jo pols, oft dy regelmatich is of ûnregelmatich, no, dan fiel ik in ûnregelmatige pols. En ja, hy is inequaal, neame we dat dan, of equaal. Mar yn jo gefal is dy inequaal, wat ynhâldt dat dy net elke slach krachtich is of like krachtich is.
Oei, dat klinkt net sa moai.
Nee, dat klinkt helemaal net moai, dus ik bin bliid dat jo noch prate.
Dêr ferbaas ik my ek noch oer, ja.
No, dan lústerje ik even nei de longen. Meie je even mei de mûle iepen goed ynademje. Even goed suchte, ja, hiel goed. No, dêr hear ik eigentlik gjin bysûnderheden oan, normaal vesiculair ademgeruis, gjin bygelûden.
No, gelokkich mar, dat moast der ek noch mar ris bykomme.
Ja, presys. Dan fiel ik even oan jo hannen. No, dy binne toch wat switterich en in bytsje kâld. Dan meet ik de bloeddruk. No, dan pomp ik him op, en dan lústerje ik even en dan mjit ik in bloeddruk fan hûndert oer sechstich. Dat is ek net al te heech. Binne je noch duzelich?
Ja, ek, ja, dêr ha ik ek lêst fan, ja.

Ja, dy sjoch ik ek, ja.
Ja. Sjogge je se no ek?
Ja, ik sjoch no ek oeral stjerren, ja.
Uh, dan, uh, sjoch ik even nei jo hals, meie je de holle even in bytsje skeef hâlde. Dan sjoch ik nei de sintraal veneuze druk, no dy ader is toch wat opset. Uh, en dan sjoch ik nei de capillair refill, dan druk ik dêr mei twa finger op jo borstbeen, it sternum. En dan hâld ik him fiif sekonden fêst, lit ik him los. No dan tel ik mei. no, dan tel ik toch fjouwer sekonden. Ik lústerje nei it hert, ik hear in S-één, S-twee, in systolische souffle, graad twa út seis. Út seis. en, even sjen hear, ik hear him foaral oan de apex. Dus it puntemaksimum is oan de apex. Uh, ik gean even nei de búk. Ik sjoch in pulserende zwelling midden yn 'e búk. Ik lústerje mei de stetoskoop, en dan hear ik oer dy zwelling in souffle. Dus, ja, ik fertink jo toch fan mooglik in hertynfarkt, in longemboly, en mooglik in skuorke yn in aneurysma. Dus ik gean no de ambulânse beljen.
Oei, ja, dêr wie ik al bang foar, want ik sjoch oeral stjerren, en ik fiel oeral oaljefanten, dus, ja.

Oei, oei. Net bêst.
Dus dan belje ik even de meldkeamer, en ik oerlis even. Wolst dat der ek op ha? Is miskien wol handich. Ja, uh, mei húsarts. Ik ha hjir in pasjint en ik ha in A-ien rit. No dêr en dêr, en ik wol him graach nei dat sikehûs ha, want ik fertink him fan in geruptureerd aneurysma en in hertynfarkt, dus ik wol dat jim no. De kontrôles binne in saturaasje fan fiventachtich prosint, in hertfrekwinsje fan hûnderttweintich, uh, en in bloeddruk fan hûndert oer sechstich, dus ik fyn him yn aardige. Hy praat noch wol tsjin my, mar it kin elk momint gebeurd wêze. Wêze. ja, se ride? fijn. dan fang. Dan fang ik se op en dan sil ik him no in ynfús jaan. Ik gean jo earst even in ynfús jaan.

Ja, dus dan krije je even wat focht fan my. Uh, en dan sil ik noch even, no ja, je EMV is maksimaal, want jo prate noch tsjin my en jo reagearje gewoan op myn ferhaal, en jo fiere myn opdrachten út.
Ja, gelokkich al.
Ja, ik mjit noch even de bloedsûker. Dus dan krije je in prikje yn 'e finger. No, dan sjoch ik bloedsûker fan fiif punt seis, no, dat is prachtich. En de temperatuer, dy is seisentritich punt sân, ja en dan sjoch ik nei jo hûd, dêr sjoch ik toch wat in bleke, grauwe man, mei wat swit op 'e foarholle. En hjir en dêr wat reade plakjes dy't net fuort te drukken binne, dus dat lykje petechiën. En ja, ik sjoch dochs ek marmering fan 'e hûd.
Oei, dat is net sa moai, nee.
Nee, nee. Oh, je fingers wurde ek al wat blau en je lippen wurde al wat blau en je tong wurdt al wat blau, dus dat is sintrale cyanose. Ja, dus no, de ambulânse is ûnderweis, dus dêr bin ik wol bliid mei. Mar, no, jo krije even wat focht fia it ynfús.
Ja, wat focht, ja ik krij ek wol in lyts bytsje toarst, dus in bytsje focht, dat soe wol noflik wêze, ja.
Ja. Ja, en je hiene it ek benaud, net?

Ja, je krije ek noch even in puffer. Want ik sil it soerstofmasker pakke. Want dan gean we even fernevelje fia it soerstofmasker en dan krije je wat long verwijdende medikaasje, sadat je toch wat mear lucht krije kinne.
Oh, gelokkich mar.
Ja. Sjoch, ik ha hjir noch in spray, dy krije je ûnder de tong, dêr kinne je wat pineholle fan krije. Mar dan meie jo de tong even omheech dwaan. En dan spray ik even. No, hè, want dat hert kin dan ek wat mear bloed krije.

Ja. Ik ha hjir noch trije tabletsjes, dat binne bloedverdunners, dy meie je no ek noch even nimme mei wat wetter. Hè, want dan streamt it bloed ek wat makliker wer troch jo faten. En, no, de bloeddruk is, ja, dan moatte je net te folle spray ha, want oars dan sakket de bloeddruk wer te fier.
Ja, dat moatte we ek net hawwe, nee.
No, en dan gean je toch mar nei it sikehûs, dan moatte we toch mar sjen oft we hjir wat oan dwaan kinne.
Ja, dat hoopje ik al. Ja.
Ja, en as je dan wer weromkomme, no, dan tink ik dat ik jo mar nei de kardiolooch stjoer, want dan moatte we toch ris even dy famyljegeskiednis, hè, je binne toch wol belest mei de famylje, mei hert- en faatsykten.

Dat we dat toch ris even útsykjen gean.

Ja, je krije fan my wat pufkes.

No. Oh, sorry hear. Ja. It iene pufke is om de luchtwegen wat wider iepen te setten, dan kinne je it slym ek wat makliker ophoastje, en dan binne je ek wat minder benaud, en dy meie je fjouwer kear deis nimme. En dan krije je in foarsetkeamer, en dan moatte je dat masker op 'e holle sette, en dan ien kear puffe, even fiif kear ynademje, en dan noch in kear puffe, en dan wer fiif kear ynademje. Hè, en dan sit der sa'n flapperke, en as dy flapperet en wat gelûd jout, dan ademje jo op in goede manier.

En dan ha ik noch in pufke, en dat is de ontstekingsremmer. En dy foarkomt eigentlik dat je ontstekingen ûntwikkelje, en dy moatte je elke dei nimme.
Elke dei. Tsjong. Mei dat masker.
Ja. No, dat wurdt even by de apoteek útlein. En it risiko dêrop is dat jo wol in skimmelynfeksje yn jo mûle krije kinne, dus jo moatte nei elk pufke wol even goed de mûle spiele.

Want as je wite plakken yn 'e mûle krije, hè, en reade slijmvliezen en it begjint wat sear te dwaan, dan moatte jo oan 'e belle lûke en dan krije je in nystatinekuerke tsjin de skimmel yn 'e mûle.
Ja, sa, ja. Want meastal as ik net drink en sigaren oan it drinken bin en in snúfke en alles derby, no dan fyn ik yts fan in stikje brie faaks ek noch wol lekker, mar mei dat dan noch wol?
Sorry, wat is dat?

Oh, gelokkich, gelokkich.